Goeiemiddei.
Goeiemiddei, wolkom werom helaas hjirre. Ja.
Ja, dit is wol in domper, hè. Ja, dit hie ik hielendal net oankommen sjoen.
Nee, jo tochten, it is klear.
It like earst sa goed en ik fielde my goed en ik fiel my noch goed. En no ha jim dan dochs wat sjoen, dus ja, it sil wol sa wêze, mar ja.
Ja, we seagen by de CT-scan inderdaad wat plakjes op de lever.

Uh, dus dat sjogge we helaas faker.

Is dat ek sa?
Nee, sjoch. Wy ha sjoen, uh, no ja, dat witte we noch net helemaal by jo, mar uh, hè, jo hawwe darmkanker hân en fanút dêr is it nei de lever ta gien. Hè, dus dit komt út de darmen wei. En de minsken wêr't jo it oer hawwe, dêr is it ûntstien yn 'e lever, teminsten faak
Ja, dat freegje ik dan net, hè, mar dan.

Ja, mar dan is it wol in oar ferhaal tink ik.
Hè, mar dat betekent wol dat it wol sich, no ja, ferspraat hat yn jo lichem.

No, dat betekent dat it fierder gien is as.
As de darm sels?

En dan, ja. En dan is de lever it earste plak, mar as je de lever, ja, dan sit it toch ek yn it bloed en dan giet it troch je hiele liif? Of?
Nee hear, it giet fanút it bloed, kin it wol nei oare, ja, hoe sil ik dat no ris even útlizze, hè, dat is mear fanút de lymfefaten, dat it dan fanút de lymfeklieren komme kin.

Ja, sjoch, it kin fanút de darm en de lever wol rjochting it buikvlies gean.

Hè, mar dat is by jo net it gefal.
Oh. Nee, geunstich.
Hè, en jo soene, dêr kinne we faak ek net safolle mear oan dwaan.
Nee.
Hè, mar de lever soene je gemoterapy krije.
Oh, gemo. Ja.

Ja, mar der binne ek operatyf ek oare dingen mooglik. Mar we moasten
Oh ja, ja. Ja, oh ja. No ja, ik stel mar in fraach, ja, as jo sizze fan it is miskien better om it mei gemo, want it is noch mar in bytsje, hè, it is net nedich om dy hiele lever derút te heljen.

Miskien is der noch, of in stikje fan de lever miskien.
Nee, it sit ferspraat oer de, oer de hiele lever.

Helaas.

Nee. Oh, dat kin net.
Nee. Dus dêrom is it toch wol belangryk om de gemoterapy te jaan, ja.
En dêr kinst it dan wol hielendal wer mei fuort krije?
Ja, dat is.
Of? Ja.
Nee, hè, we kinne it ferminderje. We sjogge ek dat it helemaal fuortgiet.
Ja. Dus it kin alle kanten út sis mar.
Ja, hè, dus we moatte echt sjen hoe't it lichem reagearret
Ja, mar dit hiene we ek noch, dit wie ek net foarsein, dat it wat sabotearje soe, no.

Dus uh, hjir hie ik ek net op rekkene. Dus no, mar ja, it kin aanst ek in kear de goeie kant oer gean.
Ja, sjoch, as de gemoterapy goed helpt en it is in folle lytseren en it is mar in lyts diel fan de lever, dan soene we noch in operaasje dwaan kinne.

Is dat in foardiel? Sizze jo?
Uh, nee, dat is net in foardiel.
Oh, dat ferstie ik dan ferkeard seker.
Nee, hè, it hat in soad bywurkingen.

Hie se, en de measten wurde der faak ek wol hiel mislik fan.
Och, dus. Och, heden.
Ja, ja.
Ja, mar dêr is miskien ek wol wer wat foar op te lossen? Ik ha ek wolris heard dat se dan helemaal yn in frieskist ofsa, mei de holle helemaal kâld en dan bliuwt it hier wol.

Kin dat ek? Of is dat.

Coolpack ofsa? Ja.
Folgens my. Mar by dizze helpt dat eigentlik net.
Oh, dus dat, oh. Gemo is net gemo. Ik tocht alles, as it gemo is, dan is it altyd itselde. Nee, dat is dus net sa.
Nee, alles wurket krekt wer op in oare manier.
Oh, is dat dan de, dat je dan mear fan in bepaalde stof brûke?
Ja, it is net de hoeveelheid, mar echt de wurking.

Ja, hè, alles wurket krekt op in oare manier en der binne in oantal gemoterapyen, dy soargje derfoar dat alle hiersellen, no ja, deagean sis mar. En by de oare is dat risiko wat minder grut, en as jo dan in coolcamp derby dogge, dan

Nee, mar dit is dus ien fan de swierdere foarmen fan gemo en dêr wurdst bêst siik fan. En is dat dan alle dagen? Of is it ien kear yn 'e wike? Of?

In hiele dei?
Dat is, no, je moatte dêrfoar in dei nei it sikehûs komme. Uh, ja, dan moatte je, earst komme jo op de poly by de ferpleechkundige en by de onkolooch. Hè, dan gean je yn gesprek, moatte je even bloedprikke om te sjen fan hoe sjogge de bloedwaarden derút en kin it lichem op dit momint de gemoterapy oan?
Oh ja, dat hie ik ek wolris, ja. Ja.

En de earste kear sille we even sjen, hoe reagearret it lichem derop?
Mar dat is in ynfús?
Ja, dat komt fan it ynfús inderdaad. Uh, en nei dy seis wiken soene je troch kinne mei gemopillen. Mar dat hinget der even fan ôf.
Dat kinst gewoan thús dwaan?

Dat hinget der even fan ôf hoe't jo reagearje op uh.
En, en, as it allegear plakjes binne, kinne je dat dan ek bestrielje? Of is dat in hiel oare foarm? Dat kin echt net?
Ja, dêr binne it te folle foar inderdaad, ja.

Ja, en dêrmei krije je it noait helemaal fuort fan binnenút bestriders, ja.
Oh, sa ja.

Ja, dat is uh.
It is in hiele swiere, ja.

No, dat is in, echt in domper, ja.
Ja, dat giet wol wat betekenjen
Ja, as ik dan mar hè, hè, as je neat dogge, dan komt it tink ik ek net goed, hè?
Nee, nee, seker net. Dan, hè, as we niks dwaan soene, dan soene je úteinlik komme te oerlijen troch de sykte. Ja.

Nee, en je ha altyd in keuze.
Ja, mar ja, dit, tusken dy trije, sjoch, ik ha ek noch net de leeftiid dat ik no tink fan it is wol bêst west. genôch.
Nee, presys.
Ik wol noch wol in pear jier mei sis mar.
Ja, no, dêr gean we seker foar

No ja, mar dan, en hoe moat ik my dêr no op tariede dan? As it sa'n, sa'n heftige trajekt wurdt?
Ja. Jo krije ek noch in ôfspraak by de ferpleechkundige op de poly, dy giet jo spesifyk oer dizze kuer noch wat mear fertellen.

En is der ek wat fan in lotgenoategroep ofsa?

Hè, want dy tinke nei in skoftke ek fan no, komt dy mislike frou wer oan. Mar ja, dy oaren begripe it dan better, dus
Ja, seker. Nee, dat is in goed idee tink ik.

Ja. En uh, de mislikheid, dy moat eventsjes oer, hè. Dêr kinne we ek wol wat medisinen tsjin jaan dus dat binne ek dingen om je op foar te bereiden. want je wurde ek siik fan fêste dingen.

Dus miskien gean jo der dan ek wol hiel goed.
Ja, oh, dy kinst al yn it foar nimme? Ja, dat is ek wol in moaie. En miskien moatte je it ytpatroan der ek op? Want ik hie eins, ik iet no wer gewoan sa as altyd. Dus dêr wie fierder neat te rêden, en no, ja.
Ja. Nee, it is, ja, júst belangryk om dêr net te folle oan te feroarjen, leit deroan hoe't je ytpatroan is.
Ja.

Hè, by de mislikheid, dan kin it wolris wat minder wurde.
Ja, ja. Dan wolle je miskien net safolle ite, nee. Nee, no ja.
Nee, mar dat is júst belangryk om dan wol.
Ja, om dat dan wol, je moatte natuerlik wol de enerzjy binnenkrije.

Mar dêr sille ek wol wer drankjes of

En ik hearde ek wolris mei gemo, dat se dan earst hiel siik waarden en dan nei in pear dagen, dan knapt it wer op.

Oh ja. Ja.
Sjoch, dat soe ek wol moai wêze.
Ja, mar dit is wol in gemo dy't je elke wike opnij krije.
Oh ja, dan sit dat der net yn, nee.

sa'n bytsje, dat it wat op en del giet. Fan krekt nei de gemo giet it earst wat.
Kloppet, de earste trije dagen sjogge we dat jo faak wat siker fiele en dêrnei, in pear dagen, dan giet it wol wer.

En dan moatte je wer, inderdaad.
Ja. Mar hoe, wat seine jo no, seis kear of?
Ja, seis wiken. En dan ien kear yn 'e wike.

Ja, ik moat it allegear even opskriuwe, want oars dan uh.
Ja, jo krije ek noch alles op papier hear, ja.
Oh, dat is fijn. Moai.
Ja, en fierder, it pasjintedossier, dêr komt it allegear yn te stean.
Komt it ek allegear yn, no, moai regele.

Dat is ek wol wer moai, dat je yn dizze tiid libje.
Ja, seker. Mei goeie ynformaasje. En der stean ek in oantal websites by, hè, wêr't je eventueel ynformaasje noch opsykje kinne.

En dan is it allegear, nee presys. Dat is ek wol fijn.

Oh ja, dat is ek belangryk, ja. No, moai. Tankewol.

No binne we útpraat.
Ja, binne wer útpraat.